Goeiemiddei.

Ja, ik ha wat ferskillende klachten wêr't ik echt lêst fan ha. Want ik ha de lêste tiid, bin ik hiel bot siik. As ik wol bewege, dan is dat muoilik om, no ja, dêrmei te begjinnen. En ja, dêr, no, irritearje ik my wol wat oan.
Ja. Jo binne wat mear stiif sizze jo.

En op welke mominten ha jo dêr lêst fan?
No ja, as ik, ja, ek gewoan by it bewegen sels merk ik hiel erch dat ik wat stiif bin, mar as ik út bêd kom en dan moat ik, no, dat giet krekt.
Ja, it oereinkommen ek?
Ja, dêr, dat wol net helemaal, dan moat ik even uh, it kostet my in hiel soad muoite.
It kostet jo muoite, oké. En hoe lang is dit al geande?
Uh, no, it is no in pear, de lêste moanne, in pear wiken, wurdt it steeds mear.

Ik ha der steeds mear lêst fan.

Ja. Ja, foaral mei it rinnen ha ik der in hiel soad lêst fan, dat ik merk dat ik net helemaal mear lekker rin.
Oké. Hé, en as jo sa sitte, ha jo dan ek lêst fan dat jo hannen trilje of dat jo dêr tremoaren dêrfan hawwe?
Ja, ik kin, mei beide hannen ha ik der wol echt lêst fan en ek mei it skriuwen, dan, dat lukt dan hast net.
It skriuwen wol ek al hast net mear.
Nee, dan kinst hast net mear lêze wat ik probearje op te skriuwen.
Dan wurdt it hiel lyts tink ik, hè?
Uh, ja.

Mei it sliepen? Uh, ik kin jûns, even sjen hear, no, ik sliep oerdeis ek wat mear omdat ik hartstikke wurch bin no telkens, omdat ik it soms muoite kostet om te bewegen en jûns uh, bin ik hiel faak wekker, omdat, dan moat ik nei it toilet, moat ik pisje.
Dus yn 'e nacht moatte jo faak pisje?
Ja, nachts moat ik faak pisje.

Nee, dan koe ik gewoan trochkoese de hiele nacht.
Ja. En even in gekke fraach, mar hoe is it mei it poepen?

Dat wol ek net sa goed.

Nee, nee. Uh, even tinke hear, want jo sizze fan goh, ik ha steeds mear lêst fan it stean en it rinnen en uh, as jo stean, hè, en jo wolle gean rinnen, bliuwe jo dan ek, ha jo dan ek it gefoel dat jo bliuwe plakken oan de flier?
Uh, ja, ik kin net mear like grutte stappen sette dy't ik earst altyd die, dus it wurde in bytsje babystapkes no. Ik ha it idee dat ik se net mear goed omheech krij.
Nee, nee. Oké. Uh, no, dat is al in hiel soad ynformaasje, hè, wat jo oan my jouwe. Merke jo ek oan it gesicht, of teminsten, as ik sa nei jo gesicht sjoch, dan sjoch ik ek dat it wat in oare, teminsten, want in strammere útstraling hat. Wurdt it wolris faker tsjin jo sein?
Ja, de bern hiene ek al sein tsjin my dat ik de lêste tiid net mear hiel levendig derút sjoch mei myn gesicht, omdat ik net sa'n soad beweging mear kin krije.

Uh, no ja, ik bin wol in pear kilo's lichter wurden en ik wit ek net sa goed hoe't dat kin, dus ik, ja, ik wit it ek net sa goed.
Nee. Uh, ja, op basis fan wat ik no sjoch en wat ik fan jo hear, fyn ik it eins ek wol wat passen by Parkinson. Sykte fan Parkinson. Kenne jo dat?
Uh, no, kinne jo wat mear deroer fertelle?
Ja, de sykte fan Parkinson is in neurologyske sykte wêrtroch't je, no, in stoffetekoart ha yn je hersenen, en. En dat hjit dopamine. en uh. En uh, no ja, dat makket dus dat jo stram wurde, stiif, de gelaatsútdrukking minder wurdt, uh, muoite ha mei it rinnen, op gong komme, of júst op 'e rin reitsje kin ek. Hè, dat jo oan it rinnen binne en dan net mear stopje kinne. Ha jo dat wolris erfaren?

Dat net, nee.
No ja, it hat dus syn útwurking op bijvoorbeeld it ekstra switten, faker yn 'e nacht pisje moatte, dat it poepen net goed wol. Dat hat allegear dêrmei te krijen.
Oké. En hoe kin ik dat krigen ha dan? Of is dêr gjin oanlieding foar?
Ja, ik wit net, watfoar berop hiene jo froeger?
Ik wie froeger boer.
Oh ja. Ja, sjoch, dat soe bêst kinne. Ha jo dan ek mei bijvoorbeeld uh, dat jo froeger gif, hè, ûnkrûdbestriding diene mei bepaalde giffen? Want dat soe ek, dat hat faak wol in oarsaak, dat kin in oarsaak wêze, it kin net ien op ien, mar it soe, it hat wol mear kâns dat jo dêrtroch it oprûn binne.
Dus it komt wol echt troch myn berop soene jo sizze.

No, wol minder en net sa goed mear de lêste tiid.
Net sa goed mear, nee. Nee, nee.
Mar kom ik hjir noch wol fan ôf?
Jo komme fan de Parkinson, komme jo net mear fan ôf. Nee, nee, hè, wat we wol dwaan kinne, is jo ynstelle op medikaasje. Hè, dat moatte jo deis op fêste tiden ynnimme en trochdat we dan it stofke dat jo no tekoart hawwe wat oanfolje, kin it wêze dat de klachten dêrtroch wat ferminderje. No, it is.
It wurdt wol minder dus.
It, it kin wol opknappe, mar fuort giet it net mear, nee.
En it wurdt ek net erger, of kin dat wol?
It is wol in sykte wêr't it hieltyd wat slimmer wurdt. Ja. Hè, dus, probearje safolle mooglik troch de medikaasje goed yn te stellen en tidich op de tiden dat wy jo foarskriuwe yn te nimmen, dat jo hieltyd konstant in bytsje in ja, konstante dosearring hawwe sis mar, wêrtroch't de klachten hooplik wat minder wurde.

It is yn prinsipe, is Parkinson net erflik, mar it kin wol wêze, hè, jo ha op 'e pleats wenne, miskien ha de bern froeger ek meiholpen mei it gif.

Dus it kin bêst wêze, it soe kinne, mar it is yn prinsipe net erflik.
Uh, en moat ik ek yts feroarje oan myn libbensstyl as ik hjirmei wat omgean, of kin ik gewoan sa trochgean?
Wat goed helpt, is yn beweging bliuwe. Dus bliuw goed yn beweging, doch alle dagen even in rûntsje rinne. Jo kinne yn beweging bliuwe troch fitness, troch jo spieren sterk te hâlden, dat helpt jo wol om, no ja, minder stiif te wurden.
En uh, kin der ek ûndersyk komme oer myn klachten?
Jo bedoele, jo wolle noch fierder troch in scan of yts dergelijks?

It soe, it soe kinne, hè, jo kinne noch troch in PAT-scan of in oare scan, mar op basis fan wat we no sjogge en nei jo ferhaal, liket it my wol hiel dúdlik dat jo de sykte fan Parkinson hawwe.
Dus dan is it net mear nedich.
Yn prinsipe is it net nedich, nee.
Nee, oké. En as ik mei myn, no ja, myn fysike klachten kin ik dus noch wol om by, noch wolris by de ferpleechkundige lâns, mar as ik mei myn psychyske klachten, kin ik dan fan hjirfan, aanst as ik my natuerlik oars fiel, kin ik dan ek by ien terecht? Of hoe sit dat?
Seker. jawis, hè, want jo ha de sykte fan parkinson, dat is inderdaad net allinnich lichaamlik, mar it giet op in gegeven momint ek in bytsje op jo kognitive, no, op jo brein sitten. Dus dêr kinne jo inderdaad wol lêst fan hawwe, hè, dat kin ek wêze dat nei de tiid, dat jo jûns bijvoorbeeld of oerdeis, begjinne je suver wat te hallusinearjen, dat jo dingen sjogge dy't wy net sjogge. Dus dat kin, mar jo kinne ek úteinlik in bytsje in demintsy derby krije. Parkinsondemintsy, dat kin, mar goed, no. Mar goed, no rinne we wol hiel bot op de saken foarút, hè?

Jawis, ik bin jo, hè, ik bliuw by jo belutsen, dus hè, ik tink dat it goed is dat we jo ynstelle op de medikaasje, dat we dêrmei starte en sjogge wat it dwaan giet, hè, en op basis fan hoe't jo jo dêrby fiele kinne we it bystelle, en dan monitoarje we elke moanne as dat nedich is. Seker. Hè, en dat is ek sa foar de lichaamlike klachten dy't je hawwe, wat je erfare. Dêr moatte we dan even nei sjen. Seker.
Ik, dan wit ik genôch.
No, dan litte we it earst sa.